No, goeiemoarn.
Goeiemoarn.

We soene noch even de útslaggen beprate fan de ûndersiken dy't we dien ha, dus we hienen in bloedûndersyk dien. No, jo meie wol even meisjen, mar dat sjocht der echt prachtich út. Nul ôfwikingen. Uh, gjin bloedearmoede, gjin oanwizingen foar ontstekingen. Uh, leverfunksje goed, nierfunksje goed. Sûker goed. Keurich. Dus dat sjocht der hiel moai út.
Dat is op himsels wol goed dus.
Dat is hiel goed nijs. Uh, dêrneist hienen we noch even de ûntlêsting op kweek setten om te sjen, sit der toch stikem in baktearje of in firus yn 'e darm? Mar ek dêr is neat út kaam. Hoe is it no mei de klachten?
No, dy binne eins wol itselde bleaun hear.
En wêr ha jo op dit momint uh, it measte lêst fan?
Uh, no, soms tink ik, ik moat nei de wc en dan gean ik, en dan hoech ik net. En in oare kear, dan moat ik der hiel gau hinne en dan is de ûntlêsting hiel tin. Soms tink ik, no sitte je mar, it liket wol ferstoppe. Dat ja, ik. Ja, en dan lûkt it wat hjir en dêr en soms tink ik no, ik koe wol ploffe. En dan, ja, ik kin it mar min ûnder wurden bringe allegear.
Nee. Ha jo in protte lêst fan gasfoarming?

Ha jo de yndruk dat as der mear gas is, dat jo mear pinebúk ha?

De iene kear bin ik gassiger as de oare kear, mar ja. No ja, dat is it ûngefear.
Ja. En foarrige kear seine jo ek al, hè, fan ik kin eigentlik net echt oanjaan fan uh, dat de klachten tanimme nei iten of júst sûnder iten, uh, as it better wurdt nei de wc gean of net.
Nee, nee.
It kin der samar wêze en it kin der dagen wêze, it kin der dagen net wêze. Der is eigentlik gjin peil op te trekken.

Nee.

No, mei de ûndersiken dy't we dien ha en dit ferhaal, dan komme we eigentlik út op in prikkelber darmsyndroom.
Dat is toch foar froulju?
Nee, seker net.
Oh. Ik tocht dat it in frouwekwaal wie.

It komt by mannen en frouwen foar. It komt wol faker by froulju foar.

Dus twatredde froulju, ientredde manlju.
Is net hielendal gek wat ik sis.
It is net hielendal gek wat jo sizze, mar it komt seker ek by manlju foar.
En wat hâldt dat yn, prikkelbere darm?
No, prikkelbere darmsyndroom hâldt yn sis mar, der is in ûndersyk west en dêrút blykt dat dy minsken ha in gefoeligere darm. As we in ballontsje opblaze soenen sis mar, dan ha jo dat de measte minsken, dy reagearje bijvoorbeeld as er tot tsien opblaasd wurdt, dan sizze se fan huh, dit fielt hiel ferfelend. Mar minsken mei in prikkelbere darmsyndroom, dêr is by fiif, fielt dat al hiel ferfelend. En dat is dus net dat jo jo oanstelle, dy darmen dy reagearje wat sneller en wat fûler. Uh, sadra't dêr wat in foarm fan útsetting is, dan reagearret jo búk dêrop. En uh, dat is hartstikke ferfelend. En it ferfelende is ek sis mar, dat we dêr net ien goede behanneling foar ha. En we sjogge faak mei in prikkelber darmsyndroom dat it troch de tiid hinne wat op en del giet. Soms giet it tiden goed, it kin ek wol maanden goed gean sis mar en dan opiens is der wer wat. Wer wat. wêrom witte we net. dan. Dan sizze minsken, komt it troch stress? No, jo krije net in prikkelber darmsyndroom fan stress, dat ha jo of dat ha jo net. We witte wol dat stress net meihelpt, dat it de klachten, as se der binne, seker wol ferergerje kin.

Uh, mar dat hoecht net. Uh, en we witte dat sis mar, sa't ik krekt sei, dat as dy darm wat útset wurdt, dêr ha jo foaral lêst fan en dat is mei gasfoarming. Dus soms kinne jo mei it iten, troch te letten op dingen wêr't in protte gas troch foarme wurdt sis mar.
Ja, uh, mar is der in medisyn foar?
Nee, dêr is gjin medisyn foar.

Ja, mei it iten. No moat ik der earlik bysizze dat sis mar, ik lis minsken altyd út oer it fodmap-dieet, dat gean ik jo sametien ek útlizzen. Uh, hiel folle minsken ha dêr baat by. It hinget der ek in bytsje fanôf hoe't jo mei it dieet omgean. Uh, fyftich tot santich prosint hat dêr in goed resultaat op. Mar dat betekent dus ek dat it net foar iderien.

Nee, seker net flau iten.

Dus, sjoch, we ha hjir in list mei dingen. Uh, wat. Fodmap sis mar, dat is eigentlik binne dat produkten dy't in protte gas jouwe. We witte allegear wol sipels, koal.

En beannen sis mar. Dy binne bekend. Mar dy list is folle uitgebreider. Ik moat earlik sizze, doe't ik dy list foar it earst seach, tocht ik dit is net bêst. Der stean apels op, ik bin dol op apels. Ik tink, dan mei ik noait mear apels ha. Dat is ek wat. Uh, der binne twa manieren wêr't jo mei dizze list omgean kinne. Uh, sjoch, hy bestiet út in reade kolom en út in griene kolom. Reade kolom, uh, jouwe in protte gas, de griene kolom net. Dus de griene produkten soene better foar jo wêze dan de reade produkten. Dus uh, jo kinne sizze goh, ik gean ris in maand lang allinnich mar griene produkten iten en hielendal neat út de reade list. En ik sjoch ris hoe't myn darmen dêrop reagearje. Mar sa't jo sjogge, dy reade list, dêr stiet nochal wat op. Dat betekent gjin gewoane bôle mear, mar speltbôle. Moatte jo mar krekt lekker fine. Dus gjin apels mear. Uh, gjin tarwe. Uh, ja, it giet frij fier. Der binne ek minsken, dy sjogge sa'n list en dy krije in soart panyk want dy tinke, dit kin noait. Uh, in oare manier om dermei om te gean is sjen fan hé, wat sit der no yn dizze list. En stean der no yn dy reade kolom produkten wêr't ik echt in protte fan krij en soe ik dy ek ferfange kinne troch yts wat yn de griene kolom stiet? Dus as ik dit sa sis, wêr neige jo it meast nei?
Ja, we moatte it mar ris probearje dan.
En soene jo dan, tinke jo dan, ik gean it gewoan probearjen en ik gean der folledich foar? Ik gean allinnich noch mar griene dingen iten? Of sizze jo, no, ik gean earst ris sjen oft ik yn 'e reade kolom in hiel soad dingen ha dy't ik yt, dy't ik ferfanger kin troch in grien yts?
Uh, ja, ik tink dat ik dat besykje.
Dat jo dat earst ris besykje.
Ja, ja.
Uh, dan is de kâns op sukses wol wat minder grut dan wannear't jo it folledich dogge, mar it kin al wol uh, helpe.

Dus, en dat, mar dat moatte jo dus, dat moatte jo erfare. Uh, hielendal klachtefrij, wit ik net, oft jo dat wurde. Mar ik hoopje dat it wat better wurdt as no.

Wol hûnderttweintich. Dus.
Dat is wol hiel âld, hè?
Dat is wol hiel âld inderdaad, mar it is volstrekt ûngefaarlik mar wol ôfgryslik ferfelend.

Uh, ha jo hiele hevige pinebúk, dan kinne jo natuerlik parasetamol nimme. Uh, dat wurket, by búkklachten is parasetamol feilich. Uh, middelen as ibuprofen en en voltaren, dy't jo sa keapje kinne by de drogist, dy binne foar búkklachten eigentlik net sa geskikt. Want dy kinne it júst wer ek ferergerje. Dus tinke jo fan, want soms, dy darmkrampen dy't by dy prikkelber darmsyndroom ûntstean, dy kinne echt hiel heftich wêze. Ik ha echt wol pasjinten hân dy't letterlik dûbelklapten fan 'e pine. Dat is lang net by iderien sa. by sommige minsken fielt it gewoan ferfelend, dy fiele de hiele dei dat ik in búk haw. No ja, dat is net normaal. Dat is net normaal. Dat fiel ik net, dat ik dy haw, sis mar. Ik wit wol dat er der is, mar ik fiel him gelokkich noait. En ha jo echt fan dy perioaden dat it echt hiel heftich is, nim dan in oantal dagen trije kear deis twa parasetamol. Uh, want parasetamol is foar darmkrampen en dat is wat dit is by it prikkelber darmsyndroom, de bêste pynstiller dy't.
Oké.
Mar jo moatte him dan eigentlik wol in pear dagen echt even op fêste mominten ynnimme. It ferfelende is nammentlik dy darmkrampen, dy komme. Dy binne hiel heftich, mar dy heftichheid is ek faak gau-achtich wer fuort.
Dus as de parasetamol begjint te wurkjen, dan uh.
Dan is it ek alwer oer sis mar. Dus as jo tinke, ik sit yn in minne perioade, dan soe ik dy gewoan even in pear dagen standert ynnimme.

Ja, dat bliuwt der wolris by.
Ja, dus. En dan sitte we echt oardel tot twa liter deis. Uh, alkohol telt net mei. Dus dat meie jo yn 'e oardel tot twa liter net meitelle.
Oké. No, ik drink gjin alkohol, dus.
Sjoch, dat skeelt in hiel ein. Mar kofje en tee mei allegear.

Dus der is gjin inkeld ûndersyk dat oanwiist dat uh, kofje bijvoorbeeld, it wurdt wol sein, dan moatte je gjin kofje drinke, mar ik haw net oantoane kind dat dat ynfloed hjirop hat.

Uh, itselde jildt, want jo gean natuerlik straks googlejen as jo thúskomme, prikkelber darmsyndroom, wat moat ik allegear net ite. No, dan komme jo tsjin dat varkensfleis wol slecht is. Blykt ek út gjin inkeld ûndersyk. Fodmap is wol bewezen yn ûndersyk dat dat echt wol helpe kin. Uh, en as jo sizze no, it befalt my hiel goed, der binne tsjintwurdich sels al resepteboeken.
Oh, tuurlijk. Ja, dan helpt dat ik op 'e tiid dêrop ynspring, ja.
Jawis. Dus, en dêr stean bêst wol lekkere resepten yn, dus as jo tinke hé, dit is inderdaad wat my helpt. Mar ik soe earst gewoan ris mei dizze list begjinne. Dy krije jo fan my mei. Ik kin him jo ek wol maile.

As jo dat leaver ha.

Ja? En dan kinne we, kinne jo dêr ris mei oan 'e slach. Mar dêr binne meardere mooglikheden. Jo kinne it sa uitgebreid meitsje as jo sels wolle.
Ik, we besykje it. En as ik tink fan oh, no kom ik wer yn sa'n rite, dan sil ik parasetamol nimme, dus.

Och, mar ik hie fan alles hie ik al yn 'e holle, dus ja.
Hoe sitte jo hjir no?
Ja, jo ha sein dat ik hûnderttweintich wurde kin. Dus dat is wol in opluchting. Ja. Och ja, mei dat itensieden, no, ik sied sels it measte fan de tiid, dus ik rêd my der wol mei.
No, dan hoopje ik dat it jo klachten ferlichtet en uh, dat jo wer wat nofliker troch it leven gean kinne.

Graach dien.